No, goeiemiddei blurren.
Goeiemiddei, goeiemiddei.

No ja, ik ha hiel erch pinerêch. Ik ha hiel erch lêst fan 'e rêch, ik ha uh, foaral, ik fiel it foaral hiel erch tusken de ûnderste ribben en it bil en it is sa'n twa wike ûngefear sa. It is samar ûntstien, ik ha ik niks geks dien ofsa. En ja, ik waard wekker en toen fielde ik it hiel erch. Echt rjocht nei it sliepen.
Oh, wat ferfelend. En dat is no twa wike lyn?
Twa wike lyn, ja.
En doe waardst dermei wekker?
It is bêst wol seurend, bêst wol, it docht hiel erch sear.
It docht hiel sear.
It bliuwt oansetten de hiele tiid.

Ja, hiel jammerend. Ik fiel it gewoan de hiele tiid, it stekt in bytsje. It is, ja, eameljend eins.

It is, hiel soms falt it fuort, mar it is eins wol hiel erch faak.
En do seist fan no, it sit foaral ûnderyn 'e rêch. Hè, en strielt it ek noch ergens nei ta út?
Ja, eins wol oare dielen fan it liif ek wol. Ja. As ik rêst, dan falt it hiel erch ta, mar as ik dan aktyf bin of dan efkes wer in tiidsje rin ofsa, dan ha ik der wol wer hiel erch lêst fan.
Oké, ja. En wurdt it ek slimmer dan, ast oan it rinnen bist of yn bepaalde hâldingen sitst?
No ja, it wurdt eins wol slimmer de hiele tiid. Uh, hoe langer ik beuzich bin, hoe ferfelender it fielt, mar sels wannear't ik oan it rêsten bin, nei it rêsten fielt de rêch hiel erch stiif oan.
Oh ja. En binne der ek dingen wêrfan't it better wurdt? Datst seist fan no, as ik dit of dat doch, dan wurdt de pine minder slim?

Bist in bytsje benaud datst it dêrmei slimmer makkest?

Wat seinen jo?
Hasto nachts ek lêst? Wurdst der wekker fan bygelyks?

Ja, ja. Ja, ik wit eins ek net wêrtroch't it komt, want ik bin, ja, ik bin wol hiel sportyf, dus ik bin ek wol in soad yn beweging.
Wat is dyn sport?
Ja, in hiel soad. Ik doch echt fan alles.
Ja, ja.

Hé, en strielt it ek noch út nei de skonken?
Uh, soms wol.

En ast bygelyks hoastest of prúste moatst, strielt it dan ek út nei de fuotten, of?
Ja, dat merk ik wol, ja.
Oké. Ja. No, ferfelend, hè.
Ja. Ik hie it in jier lyn ek wol, wie ek wol fergelykbere pinerêch, mar doe wie it nei trije dagen wol wer oer, en no is it al twa wike sa.

Ja, ik slik eins trije kear per dei parasetamol, mar dat hellet net sa'n hiel soad pine fuort.

Hat net genôch ynfloed op de pine? Oké. En uh, yn hoefiere beperkt it dy ek yn dyn funksjonearjen?
No ja, ik moat foar myn wurk in hiel soad autoride en as ik yn 'e hâlding sit, dan docht de rêch hiel erch sear. En dat probearje ik dus no hieltyd te vermijden, mar dêrfoar moat ik my wol hieltyd siik melde foar it wurk.
Oh, ja.
En ik kin ek net sa goed foaroerbûgje troch de pine.
Nee, nee. Dus it sporten lukt net en it wurkjen lukt net en benammen autoriden is wol in beperkende faktor sis mar.

Ja. En hast sels noch ideeën oer hoe't it komt, de pinerêch? Wat tinkst dêr sels oer?
Ja, no, ik bin wol sportyf, mar ja, it wie eins gewoan, ik waard wekker en ik fielde it. It is, ja, it fielt hast út it neat. Ik kin net echt in oarsaak derfoar betinke ofsa.
Nee, nee. Hè, want sommige oarsaken kinne wêze, hè, lang yn 'e selde hâlding stean of uh, kjeld bygelyks. Hè, mar ek wol drokte of stress. Hè, dan sjogge we ek faker dat minsken lêst ha fan pinerêch. Is ien fan dy dingen op dij fan tapassing tinkst?
Ja, dat soe eins wol hiel goed kinne. Ja, ik wit it net sa hiel goed. It is wat onderliggend tink ik, it is hiel erch, ja, it is eameljend, dus soms kin ik it ek wol in bytsje ferjitte, mar hiel faak ha ik der wol gewoan lêst fan.
Ja. No, witst, ik tink dat we dan mar ris even sjen moatte, hè, dat we de rêch even ûndersykje en sjen kinne oft ik, hè, dêr ek in oarsaak fine kin of hè, hoe't it mei dyn rêch is.

Ja, dat is goed, ja.

Dogge we dat. Prate we dan even fierder.